No, goeiemoarn.

Nee, ik hie it heard.
Ja. Ja, ik wie, wannear wie it, ôfrûne moandei by de húsarts west mei wat, no ja, ik ha al wat langer wat lêst fan klachten. De húsarts sei, ik ferwiis dy troch nei in psycholooch want dy kin mear foar dy betsjutte as dat ik dat kin. En sadwaande sit ik hjir no. Ik, ja, ik ha der foaral lêst fan dat ik my de lêste tiid wat, ja, wat suffich fiel, wat leech. Uh, negative tinzen haw ik lêst fan. Uh.
Kinst my, kinst my wat fertelle? Do seist, ik fiel my wat suffich, ik fiel my wat leech, ik ha, ik tink negativer.
Ja. Ja, ik sliep min. Ik kin nachts eigentlik net yn sliep komme, en dan as ik in kear yn sliep fal, ja, dan is it al fjouwer oere moarns en dan giet om sân oere, giet de wekker wer, dan moat ik wer oan it wurk. Uh, no ja, dan ha je noait it gefoel echt dat je útrêsten binne.
Wat silsto wurch wêze dan.
Ja, de hiele dei troch.

Ja, no ja, ik ha it idee dat ik op myn wurk net mear funksjonearje

As datst it diest, nee.

En ik kaam al by de baas doe't ik sechtsjin wie. No, earst as stazjêre begûn, opwurke, no, ik wurkje dêr al dik tweintich jier, ik ha dêr altyd in goed plakje hân, ik kin ek goed mei de baas. Ik sit no sûnt koarten ek yn 'e syktewet, myn baas seit ek, salang't it nedich is betelje ik wol troch. Dus hy is, hy tinkt wol mei mei my. Mar dat fyn ik wol ferfelend ,want ik ha dêr gewoan de wille net mear yn. En it is natuerlik wol sa, je bouwe wat kredyt op, dat is wol sa, nei safolle jierren. Mar ja, je wolle dat net allegear ynienen ferspylje sis mar.
Nee, mar ik kin my goed foarstelle dat, eigentlik fertelsto my, hè, sa fan ik fiel my eins net goed. Ik sliep min, ik bin dêrtroch hartstikke wurch. Ik hear dy ek sizzen, no, it wurkjen lukt my eigentlik net mear. Ik sit yn 'e syktewet op dit momint. Ik hear dy ek sizzen fan no ja, ik meitsje my dêr eigentlik ek wol soargen oer. Hoe moat dit sa mei de baas wat?
Ja, dat. Je merke dat je wat ôfglide sis mar. En dat, ja, in soad stress, uh.
Hé, is dit samar kaam, dy stress?

Doe is it kaam, nee. Dus ik hear dy eigentlik sizzen, it wie hiel, it gie hiel geleidelijk. It gie echt fan it iene nei it oare glide de skaal wat nei beneden.

Hiel stadich, ja. En wat, en do seist, no, ik sliep min. En bist in protte negatyf oan it tinken. Wat tinkst dan allegear?
Ja, uh, gewoan in bytsje doemdenken, sis mar. Dus dan bin ik de hiele tiid oan it neitinken fan no, datst dy te min fielst, datst net mear dysels bist sis mar, of dat oaren dy toch net, net aardich en leuk mear fine. Sis mar sa, sa giet dat wat mis, mar ik merk ek, teminsten, ik merk ek uh, dat hoe wurger ik wurd, dat ik ek hieltyd minder, no, gesellich bin op in feestje sis mar.

En dat hawwe oaren ek wol yn 'e gaten en dan sprekke se dy ek wat minder gau oan, no, dat se dy wat minder gau opsykje. Do wurdst minder útnûge foar dingen, dus do rekkest ek hieltyd wat sosjaal isolearder.
Ja, dus dyn wrâld wurdt steeds lytser hear ik dy sizzen. En ik hear dy sizzen, ik tink, no, it giet mar troch hjir ek yn 'e holle. Hé, en do bist hjir no by my, do bist hjir by de húsarts west.

Ja, no, harkje nei myn ferhaal is al in hiel moai begjin.
No, dat kin altyd, sawiesa, ja. Mar ik kin my ek foarstelle datst sayts hast fan ik ha in oantal fragen, of in oantal dingen wêr't ik it, no, wêr't ik by stilstean wol.
Lang om let is it doel dat ik gewoan wer normaal funksjonearje wol, sa't ik wie.
Ja, dat, dat kin ik my hiel goed foarstelle.
No, ik wol gewoan fatsoenlik, lekker sliepe kinne. Ik wol gewoan wurkje kinne, nei hûs gean kinne mei in foldien gefoel. Uh,
Dat is foar dy, ja.

Mar wat goed eigentlik. Dus do hast eigentlik, seisto, no, dit helpt my. Better sliepe, it wurk wer wat dwaan kinne straks, wer wat mear sosjale kontakten ha. Hé, hoe bist oan dy kennis kaam?

Ja, dat is ôfgryslik.

Ja. Ja, en uh, do silst fêst deroer neitocht ha, fêst dingen heard ha, fêst dingen lêzen ha. Wêr tinkst oan? Ik kin fan alles betinke, mar úteinlik moat it dy helpe, dus ik bin hiel benijd hoe't it foar dy wurket.
No ja, it is, wat ik online wol lês, is datst begjinne moatst mei de dingen dêr'tst in soad wille út hellest, dus dyn hobby's wer oppakke sis mar.
En lukt dat wat?
Ja, no, wit ik net. Ik tink, ien fan de hobby's dy't ik, ik mocht altyd graach lêze, mar dêr helje ik no eigentlik safolle wille net mear út en ek, ik kin myn kop der dus ek net mear by hâlde, want ik bin eigentlik kontinu wurch.

Dûnsje wat foar it skerm.

Ja. En ik hear dy sizzen, sa fan, want eigentlik seist my hiel folle, hè, sa fan, ik ha, lêzen holp my altyd. No, dat wol no even net. Uh, en do seist, no, ik ha online ek lêzen fan it helpt my om wol wer myn hobby's op te pakken. Hast neist lêzen ek oare hobby's?

Ja, dus ik lis no al in hiel skoft út 'e rûlearring. Ik bin fan it simmer operearre oan myn knibbel en ik bin, ja, no noch oan it herstellen by de fysioterapeut. Uh.
Lukt it om nei dy fysioterapeut ta te gean? `
Jawol, want, no ja, je meitsje in ôfspraak en ik kom de ôfspraken wol nei, dus dat. Ja, dat, dêr ha ik net in hiel soad problemen mei. Uh, mar it is wol in lang trajekt sis mar. No, want de fysio hat ek sein fan ja, do moatst der wol op rekkenje dat we wol in jier hjirmei dwaande binne om alles wer funksjoneel te krijen. Mar ja, dan leist der sa lang út it follybaljen en de rest fan it team, dat ûnwikkelet troch en dy wurde better. En ja, do stiest stil en eigentlik wurdst minder, want no ja, watst al dy jierren opboud hast sis mar oan, no ja, oan kondysje, oan technyk, ast dat net ûnderhâldst, dan fergiet dat.

Dus dêr sjoch ik ek wol wer tsjin op om dan aanst wer.
Wer te begjinnen, ja. Mar eigentlik, hè, want as ik dy sa hear, tink ik goh, it soe wol kinne dat der sprake is fan in depresje. Datst dy eigentlik net goed fielst, hè, dat der eigentlik wat yn dyn libben bard is. No, as ik dy sa hear, hasto in fikse blessuere hân, eigentlik fan yts wêr'tst dy hartstikke goed op diest en wat dy holp. En ik hear eigentlik miskien noch wol mear dingen, dy't dy foarhinne wol holpen, mar dy't dy no eigentlik net mear sa helpe.
Ja, kloppet.
Hé, en uh, eigentlik, wêr't we hjoed ek by inoar binne, is om te sjen fan wat binne dan dingen wêr't ik dy by helpe kin, mar ek wêr't in oar dy miskien by helpe kin en wêr'tsto dysels ek by helpe kinst.

En asto dat sa hearst, fan hé, der soe wolris sprake wêze kinne fan in depresje, wat betsjut dat dan foar dy?

Want wat makket dat heftich foar dy?
No ja, by depressiviteit, of depresje, tink ik yn it foarste plak oan minsken dy't it allegear net mear sitten sjogge en uh, dêr't it altyd reint ek al skynt de sinne sis mar, witst wol?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
Dat rekket dy, dat sjoch ik.

Nee. Dat hear ik, ja. Hé, en do seist, dêrby tink ik ek altyd oan minsken dy't der echt gjin heil mear yn sjogge, hè, dy't eigentlik tinke, it is wol klear eigentlik. Uh, ik freegje it dy al, want eigentlik hearre we dat by iderien te freegjen. It is eigentlik ek hiel normaal dat ast dy net goed fielst, dat it wol gebeurt, datst tinke kinst, hé, foar my hoecht it sa net.

En ûnderbewust, hoe bedoelst dat?
No ja, uh, ja, hoe lizze je dat út? It is in bytsje krekt of hawwe je aktive en passive gedachtes. En dan passyf hearst in soart stimke dy't seit fan no ja, hingje dy mar op, it hoecht net, mar aktyf tink ik wol fan, mar sa stek ik net yn elkoar sis mar. Dus dat binne twa
Der binne twa kanten Hé, en eigentlik, wat moai, hè, datst dat neame kinst. Want sa wurket dat ek. Uh, hast in bytsje it idee, as ik sis fan hé, der soe wol sprake kinne fan in depresje, dat hoecht net sa te wêzen.

Uh, it kin ek wêze datst gewoan troch alles wat der bard is, dat dyn, dat eigentlik wol dat sizze, hè, dat stikje yn dysels wat in bytsje de rek hat. Uh, dat dy rek der wat út is.

Dus we kinne it in depresje neame as dat helpend foar dy is, mar ast seist, dat helpt my totaal net, dat moatst net sa sizze, dan kinne we it ek ha dat mominteel gewoan de rek der wat út is. Dat de rek der wat ús yn 'e gedachten, de rek der wat út is yn it sliepen.

No, sjoch. Wy moatte foar dyn soarchfersekerder, helpt it om te sizzen fan hé, is dit in depresje of is dit it net? Mar eigentlik, wat in depresje yn syn basis is, is hé, der binne gedachten dy'tsto hast, dat binne, it leech fielen, it gefoel ha, hé, ik kom net mear ta dingen. Of datst it gefoel hast fan hé, hoe't in oar dat uh, hoe't in oar wille yn it libben hat, dat ha ik net sa mear. En it lukt my net mear om oan it wurk te gean. It lukt my net mear om oan it wurk te gean. it lukt my net mear om gesellich te dwaan op feestjes. It lukt net mear om de dingen te dwaan dy't ik altyd koe. En wy sizze, in depresje, dat kin eigentlik, is in soart fan langere perioade wêryn't minsken it gefoel ha fan hé, it giet net goed mei my. En dêr kin by hearre, foar sommige minsken, dat dat ek dus betsjut fan hé, miskien, as it libben sa is, dan wol ik dat miskien wol net. En der binne meardere manieren hoe't we dêrmei omgean kinne. Sjoch, depresje is net sa fêst omlijnd as dat, wat ik. It is net do hast in depresje of do hast it net. It is folle mear in soart, no, yn dy sin neamst it in glidende skaal nei beneden. sa fan, eigentlik watst moai sels ek al seist, hè, dat is dit eigentlik ek. Sa fan ergens op dat punt, iderien fielt sich wolris even, even beroerd. Eltsenien hat wolris it idee fan hé, it giet hjoed net goed mei my. En miskien tinkt ien dat ek wol in wike. In wike, tinkt dat ek wol twa wiken, tinkt dat ek wol trije wiken. Mar as dat sa in lange perioade is, en wêryn oftst merkst fan hé, op hiel folle plakken yn myn libben kin ik net mear dwaan wat ik koe. En as der dan ek noch gedachten by komme fan hé, ik wit net oft ik dit libben noch sa leuk fyn, dan is dat yn elk gefal in teken dat it goed foar dy is om te sjen nei hé, hoe krije we dat wer de oare kant wat op?

En ik ha natuerlik fanút myn rêchsek fan alles om uh, dêr mei dy mei oan 'e gong te gean, mar it moat ek yts wêze wat by dy past. En wat ik altyd sels it measte leau, is minsken ha sels al in hiel protte kennis en kunde, gewoan fan sichsels. Do bist hjir net, do komst hjir net foar it earst, datst noch noait wat meimakke hast, dêr gean ik fanút, want we ha allegear dingen yn ús libben dy't we meimeitsje. Uh, dus dêr hast ek wol dingen yn leard. En eigentlik seist ek al hiel moai dingen dy'tst eigentlik, dy't dy helpe of dy't dy net helpe. Dus wêr't ik graach mei dy nei sjen wol, is fan hé, wat kin ik dêryn foar dy dwaan? Mar ek, wat is foar dy wichtich?
Ja. Ja, dat is in goede fraach.

Uh, ja. Mar om it even foar mysels gear te fetsjen, haw ik eins sels wol in lyts bytsje even de macht oer, oer oft ik no in depresje ha, ja ofte nee. Ik kin der sels foar kieze om dat label derop te plakken of net, sis mar.

Ja, ja. Oké. Uh, dat is.
Hoe fynst dat?

En dat is by in protte lichaamlike dingen, is dat ek sa. Asto koarts hast, hasto koarts. Asto uh.
Ja, it is net sa, as jo in brutsen poat hawwe, dat dokter seit no, tinke jo sels dat jo in brutsen poat ha, ja of nee?
Nee, dat is krekt wat oars. Nee, dat is krekt wat oars. En sjoch, wy ha wol, dat neame we de DSM, dat is dus in manier hoe't wy sjogge nei bepaalde dingen en wêrfan't wy sizze, bepaalde psychyske dingen, dus as minsken uh, sich uh, sûn fiele of net sûn fiele, mar tsjintwurdich is it wat lêstiger om dêr hiel swart-wyt fan te sizzen, iemand hat dit of iemand hat dat.

Want in depresje stiet ek noait op sich.

Dat is altyd in gefolch ergens fan. It is net datsto, dat der ien of oare syktekym yn dy is, wat in depresje is sis mar. Nee, dat is yts dat ûntstiet troch omstannichheden yn dyn libben, of miskien in bepaalde gefoellichheid dy'tst hast fanút dysels. Uh, yn kombinaasje mei de dingen dy'tst leard hast yn dyn libben. Gedachten dy'tst oer dysels hast, wat al meitsje kin, seker yn perioades datst min sliepst, in protte stress hast, dat dat wat de kop opstekt.
Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, jo binne natuerlik ekspert hjiryn, ja, komme jo dit soart klachten faak tsjin of bin ik wol in nuverenien sis mar?
Do bist totaal gjin nuverenien. In hiel protte minsken ha op ienich punt yn hun libben, foldogge dy oan it hawwen fan bijvoorbeeld depresjes of it hawwen fan eangsten, dat se bang binne. Dat se eigentlik net witte dat se benaud binne foar wat komt der hjirnei? Of och, ik bin benaud de strjitte op te gean. Dat binne allegear eigentlik dingen dy't der ek wol by hearre. Wy sizze, it wurdt in probleem op it momint dat it dyn libben sa beynfloedet datst eigentlik niks mear oars dwaan kinst dan dêryn fêstsitte.

En uh, dan giet it der dus ek om, hé wat hast dus eigentlik ek nedich om hjir wer wat út te kommen? En foar sommige minsken is dat steun fan minsken om hun hinne, foar oaren is dat medisinen, foar wer oaren giet dat oer it hawwen fan bepaalde behannelingen, dy't gean oer hé, hoe tinkst oer dysels? Oer dysels? hoe giest dermei beuzich? Oare minsken helpt it om by wize fan ien te hawwen wêr't se elke dei in blok mei om kinne. Dat binne allegear dingen dy'tst dwaan kinst dêryn om te soargjen datst dy wer wat better fielen giest.

En uh, dat is altyd samen ek sykje, dat is tegearre ek sykje nei in manier fan hé, wat wurket foar dy? En ik ha allegear kennis en kunde yn 'e hûs om it dêr mei dy oer te hawwen.

Uh, en dêrop oanslute.
Ja, ik hear wol in soad om my hinne ek, minsken dy't oan 'e antydepressiva sitte. Mar ja, ik freegje my ôf, soe soks ek, soe soks nedich wêze? Want je hearre ek wol faak dat dêr nuvere bywurkingen by komme te sjen.
No, ast seist fan hé, dat is yts wat ik ûndersykje wol, dan kinne we it dêroer ha. Seker. Mar uh, tsjintwurdich sizze we, sizze we gauwer fan hé, it is yn dy sin belangriker om earst te richten op oare dingen yn it libben.

Dus inderdaad, hoe soargest datst wer better sliepen giest? Hoe soargest datst wer wat mear nei bûten komst? Hoe kinne we ek júst miskien dy leuke feestjes, dy't foar dy fan belang binne, hoe kinne we dy, no ja, wat kinne we dêryn dwaan? Uh, dat binne allegear stappen dy't we ek sette kinne. En asto no seist, der binne ek minsken dy sizze ja, mar ik tink dat allinnich dy medisinen it foar my dogge. Uh, dan sil ik dy ek sizze, medisinen binne ek gjin wûndermiddel dêryn. Der is, der binne omstannichheden yn dyn libben dy't meitsje dat dit gebeurd is, dus dat kinne we mei syn twaën ûndersykje. We kinne mei syn twaën ûndersykje fan hé, uh, wat tinkst eigentlik oer bepaalde dingen? We kinne mei syn twaën ûndersykje fan hé, uh, wat tinkst eigentlik oer bepaalde dingen? We kinne mei syn twaën ûndersykje sa fan hé, binne der dingen wêr'tsto eigentlik mei ompakst, wêr'tst it mei net ien oer hast? Uh, en we gean sjen nei hé, welke dingen binne foar dy wichtich?

By sommige minsken bringt dat wol wat. Mar dat is foaral ek in hiel, hiel grut stik watfoar heil sikest der sels yn?

Ja, no ja, foar sommige minsken helpt it om it beide te dwaan, mar as ik dy sa hear, mei alle klachten dy'tsto hast, uh, soe ik derfoar kieze om mei dy foaral mear te sjen nei hé, wat witst al dat wurket?
Ja. Ja, dan kinne we yn it deistich patroan sis mar, yn 'e deistich. Wêzen al dingen oanpasse.

Fia dêr.

In bytsje yn besykje te finen.
Ja, en as dat net wurket, dan binne medisinen ek wol in opsje.

Allinnich, ik soe wol sjen wolle mei dy inderdaad nei hé, wat kinne we yn dat deistich libben dwaan om dat foar dysels better te krijen. En ik leau datst der hiel goed oer neitocht hast, want eigentlik neamdest al wol in oantal dingen, hè.
Ja. Ja, mar ja, sjoch, ik rin hjir al in skoftke mei om, dus ik tink ek wol, no, fan je betinke wol in manier, mar dat is altyd dreech om, ja, om de died nei it wurd te setten sis mar.
Ja, ja. Dat snap ik, ja.
No? Want je kinne wol alle dagen sizze oké, hjoed gean ik om acht oere fan bêd en dan gean ik earst oardel oere te sporten en yt ik sûn, mar ja, as je dan acht oere de wekker ha en je binne sa wurch dat je tot tolve oere lizzen bliuwe en dan ontbijte mei in kâlde pizza fan juster, no ja, dan stiest eigentlik al trije-nul achter sis mar mei de ôfspraken dy'tst mei dysels makke hast.
Ja, en dat, en soms hè, freegje we ek wol in hiele protte fan dysels. Want eigentlik, as ik dy sa hear, tink ik goh, hoe moai is it dan datst mei dysels plannen makkest, mar ik hear dy ek sizzen, ik moat en op 'e tiid opstean en ik moat dan ek noch sûn ite en ik moat noch dit en ik moat noch dat en ik moat eigentlik noch sus en ik soe dy jierdei eigentlik noch dwaan moatte en ik soe dat noch dwaan moatte. En dat soart gedachten kinne ek hiel erch ús it gefoel jaan fan sjochst wol, ik kin it allegear net, ik doch it allegear net goed. Dus wêr't myn foarkar dan nei útleit is dat we dan mei ús twaën sjen gean nei in plan dat foar dy, no ja, dat wat minder heech ynset is.
Ja, dat is sa, mar sjoch, it is ek sa, je lêze in soad en je witte wat sûn is foar de minsk en wat net sûn is foar de minsk. Je witte dat it sûn is om in banaan te iten, mar dat it net sûn is om in pizza te iten. Je witte dat it goed is om alle dagen op syn minst in oere te bewegen en dat it net goed is om de hiele dei op 'e bank hingje te bliuwen sis mar. Mar uh, it goede is net altyd it maklike en soms ha je wol even ferlet fan it maklike. Uh, mar it is wol dreech om dêr in middenwei yn te finen of om dêr überhaupt in begjin mei te meitsjen sis mar.

Uh, ja, op it heden wol. Myn sosjale netwurk is lytser oan it wurden, wat ik sei, minsken, no ja, dan komme je der ek wol achter dat minsken eigentlik freonen binne as it goed is, mar je witte net altyd wat je oan se ha as it net goed giet. En ik ha gjin partner ofsa fierder. Gjin bern. Uh, famylje wennet fier fuort, dus, want ik bin ferhuze, myn famylje komt hiel ergens oars wei. Dus ja, dan stean je wol frij, frij.
Dan binne je frij allinnich, ik hear it jo eigentlik wol sizzen.

No, nee.

Nee, want ja, je wolle net elke kear wer oan 'e grutte klok hingje fan no ja, it giet even net sa lekker, ofsa. Soms dan freegje minsken wolris hoe is it? En dan sis ik ja, it is gewoan net in topdei sis mar. Mar dat ja, dat is it dan ek wol.
Wat soe der barre ast dat wol sizze soest?
Ja, dan ha je toch dat stimke yn 'e holle dat dan seit fan dêr ha minsken gjin ferlet fan, om dat oan 'e holle oan te hearren. Minsken wolle gewoan, minsken wolle gewoan hearre dat it goed giet en dan kinne se oer dingen prate dêr't se it sels graach oer ha wolle.
Hé, mar ien ding dy't ik as psycholooch hiel faak sis is, moatst net altyd alles leauwe watst tinkst. En wat ik dêrmei sizze wol, is dat wy gedachten ha dat wy oan dingen tinke kinne dy't ek meitsje dat we ús dus ferfelender fielen gean, dy't meitsje dat je it gefoel ha kinne fan uh, oh, dit, sjochst wol, ik misluk. Sjochst wol, oare minsken wolle hjir niks fan witte, dy wolle niks oer my hearre. Uh, wylst in hiel protte minsken, dat sei ik al, hè, dy kenne dat gefoel wol. Dy kenne wol dat gefoel fan hé, sa no en dan giet it net goed mei my.

Is wol hiel goed, ja.

Poeh. Echt hear, ja. En dat kin ik ek hiel goed foarstelle en dat begryp ik ek, uh, dus ik ferwachtsje ek echt net, witst, ast, ik kin dy hjoed hjir gjin uh, wûnderbriefke jaan mei, of ik ha gjin stafke of yts wêrmei't ik sizze kin, no en hjoed winskje ik dat foar dy alles oer is. Dat ha ik net. Dus ik tink dat we dêr mei syn twaën ek nei sjen moatte, asto dit oangean wolst, fan hé, hoe komme we dan op in punt wêryn oft minsken ek fan dy hearre meie hoe't it mei dy giet.

Ik tink, as dyn, ast by dysels tinkst fan hé, it is moarn oer, dat kin ik no al sizze, dat kin ik dy op in briefke jaan hjir, dat gean we net rêde.

Omdat, dit is ek net yn in dei kaam.

Do ferteldest my al, dit is al wat langer, wat spilet. En uh, ik kin net fan te foarren sizze fan no, sa lang giet it by dy duorjen, want dat hinget fan hiel folle dingen ôf, hè, sa fan. Mar we kinne wol mei syn twaën sjen nei hé, welke stappen kinne we wol sette? En foar sommige minsken kin it dan ek frij rap dat se sich alwer wat better fielen gean. Want soms giet dat echt om fertelle oan de minsken yn dyn omjouwing fan hé, it giet net goed mei my. Ik bin bin by in psycholooch west en dy seit toch dat ik miskien wol wat depressivich bin. En ast dat in hiel ferfelend wurd fynst om te sizzen, dan seist hé, ik merk dat ik my, dat ik hiel min sliep, dat ik my hiel leech fiel en dat it wurk my net mear lukt.

En ik ha eigentlik de minsken yn myn omjouwing no júst nedich om even wat mear uh, gezelschap te hawwen.
Ja. Ja, kloppet.
Ja. En no, ik bin ek fan mysels even oan it sjen, hè, sa fan as ik dy sa hear en as we it hjir sa oer ha, dan sjoch ik al in oantal dingen wêr't wy it yn elts gefal oer ha kinne. Dat we it ha gean oer hé, welke gedachten helpe dy, welke dingen tinkst dy't helpend binne, welke gedachten binne der dy't dat net binne? En dat we mei syn twaën ek sjen gean nei hé, watfoar dingen kinsto yn dyn deistich libben dwaan wêr'tst dy better fan fielen giest?

En dat hoege gjin grutte dingen te wêzen, hè.

Kinne we ek mei syn twaën dwaan.

Uh, want ik kin my ek foarstelle, ast sa wurch bist en ast dy net goed konsintrearje kinst, dat dan in list meitsje ek al wol.
Ja, dat is ek al in opjefte.
Dat snap ik hiel goed, ja. Hé, mar wat ik noch it meast wichtich fan al fyn, is datsto it gefoel hast fan hé, ik kin myn ferhaal dwaan hjir. Hoe is dat foar dy?
Ja, dat is wol noflik.

Jawol, ja.
Oké.
Ja, en ek wol, it is ek wol noflik om it ferhaal kwyt te kinnen by ien dy't der ferstân fan hat sis mar, no, dat je lang om let wol it gefoel ha dat je even heard wurde.
Ja, en do bist net de iennichste, echt net. It is, as ik dy sa hear, kin ik my hiel goed foarstelle. Ast eigentlik dy minsken net yn dyn omjouwing hast, dyn famylje net yn dyn omjouwing hast, datst dus eigentlik wol hiel folle altyd beuzich bist en dat wol dan ynienen net mear, dan snap ik wol dat dan de omstannichheden ek sa binne, dat je je.
Ja, en je sitte de hiele dei toch mar wer op sosjale media foarby kommen hoe leuk oft elkenien it wol net hat. No, dan tink ik wol gau fan no ja, dan bin ik de, de nuvere dertusken sis mar, de vreemde eend in de bijt.
Ja, en dat bist totaal net.
Nee.
Hé, en der is noch in rjochting wat we noch net besocht ha, wêr't we it ek noch net oer hân ha, mar dêr tink ik wol oan, hasto wolris heard fan plakken wêr't minsken byinoar komme, dy't elkoar júst ta krêft binne op dit soart mominten? En dan ha ik it dus oer bijvoorbeeld uh, de depresjeferiening hat hjir yn Ljouwert mominten yn 'e wike dat je it mei-inoar deroer ha kinne.
Der is in depresjeferiening?
Ja.
Ja, dy praatgroepen dat ken ik wol yn 'e sin fan ik ha der wol fan heard. Uh, it is yn myn holle benammen in ding dat je kenne fan films. Natuerlik. Echt Amerikaansk. Mar nee, ik ha der sels noch noait oer neitocht dat soks ek yn Fryslân wol bestean kinne soe.
Ja. It is hjir yn Fryslân ek en we ha it hjir ek gewoan uh, no, ast wolst, kin ik dy in listje meijaan, dan kinst sels thús ek even sjen oft it wat foar dy is of net.

Ja, soks soe faaks wol noflik wêze.
Ja, dat kin ik my, dat kin ik my yntinke.

Is jo ûnderfining dat minsken dêr oer it generaal in soad úthelje?

Oké.
Uh, foaral omdat oaren miskien krekt yts sizze kinne wêrfan'tst tinkst och, do begrypst wat ik bedoel. Of dat in oar sizze kin tsjin dy fan hé, uh, foar my wurket it om dit en dit te dwaan. Dêr kinne minsken in hiel protte úthelje en ik hear fan in protte minsken dat dat wol helpend wêze kin. Dus ik soe dy dat ek eigentlik wol gunne, om te fielen datst net gek bist, datsto net nuver bist. Bist gewoan wa'tst bist en do giest gewoan troch in muoilik stikje libben hinne. En dêr komt ek wol wer in wei út.
Ja, mar soks is ek wol wer spannend natuerlik. Dat binne wol wyldfrjemden, no.
Ja, dat kin ik my hiel goed foarstelle, ja. Hé, en wat makket dat foar dy spannend? Omdat it frjemde minsken binne?
Ja, nuver, ja, it binne frjemden, je kenne se noch net en de dingen dêr't je oer prate is wol frij persoanlik. No ja, as je it dêr mei je âlders en dus, no ja, de sosjale kringen, of wat derfan oer is, as je it dêr net iens mei beprate kinne, wêrom dan wol mei minsken dy't je noch noait sjoen ha?
Nee. Wat tinkst? Wêrom soenen minsken dat dwaan?
No, miskien júst omdat je dan ek net it, as jo, ja, as jo mekoars foarskiednis net kenne, dan geane je der wol carte blanche yn sis mar.
Ja. En de minsken dêr ha ek hun ferhaal, hè. It is net datsto dan fielst fan hé, ik bin, ik bin, ik bin dy persoan dy't wer mei in hiel ferhaal komt. Kom ik wer oan, nee, want eltsenien sit dêr mei dat gefoel.

En ik tink dat dat, dat kin helpend wêze. En ik kin my hiel goed yntinke dat it, dat it spannend is om te sjen fan hé, hoe kom ik dêr dan? Wat is dêromhinne? Dus wat ik sis, ik jou dy gewoan earst in listje mei wat dingen wêr'tst nei sjen kinst. Kinst deroer neitinke en wêr't we dan folgjende wike of dy wike dêrnei ris even mei syn twaën nei sjen fan hé, is dit yts watst dwaan kinst?
Ja. Ja, dat is wol in goed idee, tink ik.

Sille we dat?
Ja, dat is wol goed.

En dan prate we elke wike ôf no?
Sille we dat mar dwaan? Ja?
En hoe lang dogge we dat?
Uh, faak sis ik tsjin minsken hé, sille we elkoar yn elk gefal uh, ris in kear as fiif sjen. Dus fiif wiken, dat we elkoar elke wike even sjogge en dat we de fyfde kear ek even, en dat we elke kear wol sizze fan hé, wurket dit foar dy? Of moatte we miskien yts oars dwaan?

Dat we per kear eigentlik sjogge.
Sjen fan hé, wurket dit foar dy? En dan planne we der wol fiif yn no, dat betsjut net datst se alle fiif nedich hast of dat we dêrnei net troch kinne, mar dat we mei ús twaën sjen gean fan hé, wurket dit foar dy?

Of wurket dit net? En dêrmei kinne we dan wer fierder.
En wat moat ik tsjin de baas sizze, hoe lang oft dit duorje kin? Want dy, ja, hy sei wol fan salang oft it duorret betelje we wol troch mar ja, ik tink net dat ik der noch in healjierke útlizze kin sis mar. Op in gegeven momint tinkt hy ek, no
Litte we mei ús twaën sjen, ik soe tsjin de baas sizze, op dit momint kin ik net oan it wurk. Ik gean, ik bin dermei dwaande om dat sa snel mooglik wer te kinnen. Sûnder druk, sûnder datst metien fielst fan no, ik moat nije wike der wer stean.

Ik hear oan dy dat dyn wurk uh, dy eigentlik ek wat poaten jout om op te stean.

Ja. Ja, dêr helje ik toch ek foldwaning út, no.
Ja, dêrom, ja.

Ik gean hjirmei oan 'e slach.

Dan dogge we dat.
Moai. No.

Dan sjoch ik dy nije wike.
Is goed, oant nije wike.
Oant nije wike.